Dat is noch problematysker.
Helemaal mei inderdaad.

It petear fynt plak by de mem thús. No, we sjogge inoar hjoed foar it earst. En uh, dit petear is ek wol in bytsje bedoeld, tink ik, as kennismakking en ik wie wol hiel benijd oftsto ek wat mear oer dysels fertelle kinst, of oer dyn achtergrûn.
Ha ik in namme, of makket dat net út?

No, ik bin fiventweintich jier en ik wenje yn Ljouwert. Ik ha twa bern, de jongste. De jongste is trije en de âldste is seis. En se ha beide in oare heit, komme út twa ferskillende relaasjes. Uh, en se ha mei beide heiten mominteel gjin kontakt. Uh, ja, op it gebiet fan ferslaving, uh, tik ik ek alle boxen oan. Ik brûk drugs, drink in hoop en ik rook in soad.
No ja, ik woe eigentlik, ik stel dizze fraach omdat ik graach wat witte wol fan dyn eigen jonge jierren, sis mar. Datst wat fertelst oer wêr'tst sels weikomst, oer thús en uh, kinst dêr wat oer fertelle?
Ja, no ja, ik bin no opgroeid samen mei myn broer en uh, ús heit wie ek net yn byld. Mem hat altyd allinnich foar ús soarge en dat wie net altyd maklik. We hiene ek net altyd alle mooglikheden kwa sinten en schoolmogelijkheden dus uh, ja, no ja, dat foaral.
Ja. En uh, watfoar soart bern wiesto?
Uh, no, ik wie wol altyd in vrolijk bern, faak op de foargrûn en ja, aanwezig, ik sis dingen foardat ik neitocht.

Wiesto de âldste? De jongste?
Nee, jongste.
Hy is fjouwer jier âlder.

No, myn mem dy hold wol echt in hiele hoop fan ús, dy leafde ha ik wol altyd field. Mar ja, we binne natuerlik opgroeid sûnder heit, dus dat misse je. Der is net in vaderfiguur, in heitfiguer yn byld. Uh, mar wol in goede bân mei myn broer en mei myn mem ek, ja.

Ja, seker.
En uh, wie jim heit stoarn? Of?
Uh, nee, dy binne nei de skieding, ha dy gjin kontakt mear, ik, ja, ken him eigentlik ek net.
Do wiest noch sa lyts datst gjin herinneringen oan him hast? En uh, uh, binne dyn âlden in foarbyld foar dy? No, foar dyn heit is it dus muoilik, omdatst dy eigentlik net kennen hast, mar dyn mem?

Alle ballen heechhâlde en wurkje en ús, dus ja. Dat sjoch ik op sich wol as in foarbyld.
En uh, hie jim mem ek noch wat stipe fan har famylje? Hiene jim ek pakes en beppes en omkes en tantes?
Uh, pake en beppe wol, mar omkes en tantes net. En dêr kamen we ek gewoan wol oer de flier en dat wie altyd goed, allinnich dan wol fan myn mem's kant, oan myn heit's kant dus helemaal net.
Dêr ha jim helemaal gjin kontakt mei?
Nee, helemaal net.
En ek gjin neefkes en nichtjes?

Oh sa, ja. En uh, do, ja, do hast al ferteld datst sels behoarlik wat drinkst en drugs brûkst en ja, dat is natuerlik toch wol lêstich, dyn bern meie ek net thús op it momint, ha ik begrepen.
Nee, nee, kloppet. Nee, dat is ek wol in bytsje wêrom't ik hjir sit, want ik soe graach wer, no ja, alles wer in bytsje op 'e rit krije en myn bern graach wer thús ha wolle.
En wat is dêrfoar nedich tinkst?
Dan soe ik earst fan de middelen ôf moatte.

Stabiliteit, ynkommen, ja.
En uh, slagget dat?

Want wêrom net? Kinst dêr wat oer fertelle?
Ja, no ja, it is toch tink ik in opstapeling fan allegear emoasjes en dat probearje je dan op in ien of oare manier toch te ferdôvjen en dan gripe je toch wol gau nei middelen.
En dan, no ja, dan is dyn hûshâlden sadanich en dat kostet natuerlik ek in protte jild. En dan kinst net sels dyn bern grutbringe, wylst dat eigentlik wol graach wolle soest.
Ja, ja. Gewoan in stabiler leven, hun lekker thús en uh, gewoan oan it wurk. Ja, ik wol it ergens wol, mar ja, as je ferslave binne, ik wol my der ek net ûnder ferskûlje, mar uh, dan ja, dan giet dat wol lêstich.
Ja, dat is net maklik, nee.

Uh, no ja, ten earste tink ik dat ik foar mysels de boel op 'e rit krije moat foardat ik foar bern soargje kin, want ik snap ek dat it in ûnfeilige situaasje is om se no by my te hawwen.

Ja.
Wat is dan bijvoorbeeld ûnfeilich by dy?
No ja, it feit dat ik natuerlik in hoop drugs brûk, stean ik ek net altyd foar mysels yn. Dus ik kin soms echt hiele dingen kwyt wêze, en as der dan, ja, as ik dan twa lytsen thús ha, de jongste is trije, dat is uh.
Mar datst letter net mear witst watst krekt dien hast ofsa?

Ja, dat is net helemaal.

Nee, nee. En uh, ja, ferslavingssoarch, dat soe miskien in mooglikheid wêze kinne, om dêr wat steun by te sykjen. Hast dêr wolris oer neitocht?
Uh, jawol. Seker, ik tink ek wol dat dat de folgjende stap wêze moat, want ik, ja, ik soe ek wol graach wer oan it wurk wolle, mar op dit momint, ik ha wolris, ik ha yn 'e hoareka wurke, mar dat is natuerlik ek in, ja, in omgeving wêryn't in hoop dronken en drugs brûkt, dus ja. Ergens wol ik wer oan it wurk en ik fûn de hoareka hiel leuk, mar dat is ek wol wer in triggerpunt, dus ik tink dat it wol even saak is dat ik mei ferslavingssoarch oan 'e gong gean.
En uh, hast dêr al stappen yn set?

Want, wêrom net?
No, ik wit ek net helemaal goed wa't, hoe't ik dêr kom.

En uh, wêr't ik no, sis mar, moat ik earst nei in húsarts of moat ik, uh.
Oftst der sûnder ferwizing mooglik terjochte kinst.

Ik tink wol datst earst nei in húsarts moatst. En is dat in grutte stap foar dy, om dêrhinne te gean?
Uh, no ja, ja. Ja, mar ik bin wol op in punt dat je alles dogge foar de bern. Dus ik wol it wol graach.
En uh, ik bedoel, tusken wollen en it dwaan, dêr sit natuerlik wat romte. Betsjut dat ek datst op koarte termyn de húsarts bellest foar in ôfspraak?
Uh, no, dy ôfspraak soe ik wol mei mysels meitsje moatte, ja. Ja.

En moatst wol fertelle hoe't de situaasje is en dy kin dy dan op dyn fersyk trochferwize nei ferslavingssoarch.
No, liket my sowieso in goede.
Ik tink datst dêr in hiel soad oan ha kinst, ja.

Ja, want it kin ek hiel bot wêze, datst dan in skoftsje opnaam wurde moatst. Dus dan wennest net thús en dan, ja, dat, ik wit net krekt hoe lang oft dat trajekt duorret.
Nee, dêr ha ik ek gjin sicht op, hoe't dat.
Mar ik tink datst dan gau trije maand bijvoorbeeld ergens yntern bist, om dêrôf te kommen.
Ja. Ja, dan nei dy trije maand, silst dêr ek noch wol even wêze.
No, dan hast noch wol begelieding nedich.
Ja, ja, dan komme se, dan komme de bern earst net thús sis mar.

Dy sitte by in pleechgesin.
En komst dêr wolris?
Uh, nee, ik ha gjin kontakt mei se.
Oh, dat liket my ek wol hiel muoilik.
Ja, seker, is it ek. Mar dat is no folgens, ja, dat is ûnfeilich folgens de, de minsken.

Ja, de ynstânsjes.
Dy tinke net dat dat fertroud is datsto se ek ris even thús hast.
Nee, dat ik net, nee. Ik bin net foar mysels, en dat is natuerlik ergens ek sa, dat erken ik ek wol.
En uh, hast dêr wolris yn it pleechgesin west? Witsto wol by welke minsken oft se binne?
Nee, gjin idee, nee, helemaal gjin idee.
Och. No ja, asto, asto sjen litst datst fan goede wil bist en datst, no ja, dyn leven wer op 'e rit krije wolst en do giest sa'n trajekt yn by ferslavingssoarch, dan soe der miskien stadichoan ek ris praat wurde kinne datst se ris, no ja, ris in kear yn it pleechgesin op besite giest, om dyn bern te sjen. Hè, earst mei dy pleechâlders derby bijvoorbeeld.

Ja, no ja, dat is ek wol wêrom't ik hjir bin, natuerlik. Natuerlik. ik wol ek sjen litte dat ik it echt, dat ik no stappen bin oan. Dus ja. We ha al hiel wat hân, hè.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 En ek, yn it stikje dêrnei, ik soe ek wol graach sjen wolle, hé, wat past by my kwa wurk of miskien oait noch in kear nei skoalle of uh, ik ha natuerlik yn 'e hoareka wurke en ik tink dat it goed is foar my om dêrút, omtrint de hiele alkohol en drugs. Dus ja, ik bin ek op syk nei in soart beroepenkeuze-yts. om dêr miskien wat begelieding yn te krijen.
Datst dat, uh, datst dan in switch makkest yn dyn wurk en datst dêr mooglik ek wat oplieding foar dochst, om dêr terjochte te kommen.
Ja, as ik yts fyn dat ik leuk fyn, ja, ik ken ek net better as de hoareka, dus ja, as der ien mei my meisjen kin wat der eigentlik noch mear is en wat dêrfoar nodig is, nedich is, bijvoorbeeld, sa'n oplieding.
Mar uh, kinst ek noch wat fertelle oer dyn eigen foaroplieding? Wat hasto dien nei de legere skoalle?
Ik ha vmbo dien.

Uh, gewoan ferpleechkunde, omdat ik net wist wat ik dwaan woe. En dêr bin ik eigentlik nei in jier, bin ik dêrmei stoppe. Ja. Dus ik ha eigentlik allinnich in vmbo-diploma.
Ja, ja. En hoe wie dy oplieding fan ferpleechkunde? Wiest dêr in bytsje thús? Of wie dat wat foar dy?
No, net echt. Nee, dêrom bin ik der ek gau mei opholden. Ik, ik bin derhinne gien omdat in hoop freonen fan my dat ek dienen, in freondin fan my, mar ja, nee, ik fûn it helemaal niks.

It kontakt mei minsken wol, dat ha je natuerlik ek yn 'e hoareka, mar uh, ja, nee, ik fûn ferpleging niks.

Uh, no, ik fyn it toch, minsken yn in ferpleechhûs, uh, dy binne toch wat swakker, leger yn enerzjy, en dat wie júst itgene dat ik sa leuk fûn oan de hoareka, dat je altyd foarnaamlik blije minsken ha.

Dy't oan it feesten binne, enzovoort.

Ja, gewoan in bron fan enerzjy sis mar. Ja.
En uh, ja, yn 'e soarch, hè, ferpleechkunde is natuerlik in ôfdeling, of in stúdzje yn 'e rjochting fan 'e soarch. Yn 'e soarch binne natuerlik folle mear mooglikheden.

Soest ek noch tinke kinne oan berne-opfang.
Ja. Of ûnderwiis.

No, dat liket my wol wat, eigentlik. Ja, nee, ûnderwiis, dat is wol yts dat my altyd op in bepaalde manier lutsen hat. Ja, ik wit net wêrom. Ja, mar goed, dat is no noch net helemaal oan 'e oarder. Mar, uh.

Ja, want it is in mbo-fjouwer tink ik, hè?
Ik tink it wol.
Ja. Ja, no ja, dat soe in moaie stap wêze.
Mar ja, dat is natuerlik wol pittich, asto ek noch twa lytse bern thús hast.

Nee, nee, kloppet.

Mar sowieso, dat sil wol net genôch wêze. Ik leef natuerlik no wol fan in útkearing.
Ja. Mar ja, ik tink datst dan miskien mei de útkearjende ynstânsje prate moatst, asto leare meist mei behâld fan de útkearing, datst net hoechst te sollisitearjen. Want ik tink om en twa lytse bern grut te bringen en derby te learen, en dan ek noch te wurkjen, dat dat helemaal. Ja. Dat freget nochal wat. Ek sjoen dyn achtergrûn, hè, do moatst ek aardich noch wurkje oan dysels, om dit allegear wer wat op 'e rit te krijen. En dat giet ek net fansels.
Nee, seker net. Even sjen, hear.
Oh, dat woe ik ek noch freegje. Ik bin hjir by dy thús, mar ik, as ik hjir sa om my hinne sjoch, dan sjoch ik in hûs, uh, it is hjir reedlik opromme. Hasto genôch sliepkeamers om de bern hjir, om de bern thús te hawwen? Ik kin net sjen hoe't it hjirboven is.

Dus it hûs is op himsels geskikt.
Ja, seker.

Nee, dat is allegear op 'e fyts te dwaan. Ja. Ja, ik ha dit hûs mei wat gelok keapje kind mei wat help fan myn mem en de bern binne hjir ek opgroeid, sis mar. Dus dit is in fertroud hûs foar se.
Oh, de bern, do hast sels wol op 'e bern past?
Ja, mar se binne by my fuorthelle op in gegeven momint omdat ik te faak yn oanrekking kaam mei plysje en meldingen fan de buorren dat ik, ja, swier ûnder ynfloed wie. Dus fia veiligthuis binne dy bern toen út hûs pleatst, ja.
Heftich.
Seker, ja. Dat wie foar my ek wol, dat is no oardel jier lyn, dus ja. Ik kom no op in punt dat ik echt tink, it kin net mear.
Mar toen wie dyn jongste ek noch wol hiel lyts, doe't dat allegear gebeurde.
Ja. Ja, en de âldste is wat earder by my fuorthelle. En uh, ja, en de baby úteinlik, ja, dat wie eigentlik toen noch in baby natuerlik, mar dy úteinlik ek, ja.

Mei dyn buorlju?
Dat binne?

Ja, dy sjogge net it ferhaal derachter. Dus ik tink dat ik wat dat betreft in bytsje de gekkie fan 'e buert bin, sis mar. Ja.
En hoe is dat foar dy?
Ja, dat is wol heftich, want it komt natuerlik wol, ik brûk net samar, dus uh, it is natuerlik wol yts dat je probearje op te foljen, wat je net hawwe, dus uh, it is wol pynlik om te sjen dat minsken my dêrop beoardielje. Mar goed, oan de oare kant is dat it iennige dêr't se op oardielje kinne, dus ik snap it ek.
Ja, mar uh, as de bern net mear by dy wenje soene, soest dat, soe dat, is dat dan net hiel muoilik foar dy om sa'n persoan te wurden yn 'e buert? En it is ek wol in druk, moatst it ek wol wat wiermeitsje dan, it is miskien ek wol wer in goede útdaging.
Ja, ik tink ergens miskien is ek de druk júst wol even goed, dat je inderdaad sjen gean fan, ja, dat je it idee ha dat minsken ek in bytsje mei je mei sjogge.
Ja, dat der wat op dy let wurdt en datst it wol goed dwaan moatst.
Ja, want yn dy hiele ferslaving ha je, kwa sosjale kringen, ek net mear in hoop kontakten.

En uh, sjoch, je ha yn dy situaasje, kinst sizze der binne risikofaktoaren, hè, en de risikofaktoaren dat binne bijvoorbeeld dyn middelengebrûk, en asto dan net mear helder en ferstannich mei dyn bern omgean kinst op sa'n momint, mar hast ek beskermjende faktoaren. En beskermjende faktoaren, dat kinne ek kontakten wêze mei de buorlju, hè, dy't ek even meisjogge en dy't ris even wat foar dy opfange kinne, dy't ris even oppasse kinne, of dy't dy even bystean kinne as it even net wol.

Ja. En dat jildt ek foar dyn famylje, want jim mem bijvoorbeeld, is dat dan in beskermjende faktor yn dit gefal?

Ja. Ja, en dy fynt it ek wol hiel schrijnend wat der allegear spilet, ik ha hiel lang, dat begripe je natuerlik wol, wat stikem dien. Mar uh, ja, dat, sy is natuerlik no ek op 'e hichte fan de hiele situaasje, dus dat docht har wol hiel erch sear. Mar dy is der altyd, ja, dêr kin ik altyd op weromfalle sis mar.

Ja, dy sjoch ik wol minder troch it hiele, no ja, de ferslaving en alles deromhinne, mar as ik him sjoch, dan is it goed. Mar dy sjoch ik net mear wykliks, sa't dat wol wie.

Uh, no ja, úteinlik wol. Dat is noch net echt yts dat sich foardien hat, mar hy hat sels gjin bern. Dus uh, mar ik fertrou him der wol yn.
Ja, ja. Dus dat soe eventueel, of dy't ris in putsje foar dy dwaan in, dat helpt natuerlik ek al.
No, dat, ja, dat soe wol kinne, ja. Mar goed, dat is ek wer yts, dy bân moat miskien ek wer wat groeie.

Ja, absolút, ja.
Uh, no, wy ha it al hân oer de oplieding dy'tsto dien hast en uh, ek noch in fraach fan fynsto learen belangryk?
Learen?
Ja, om wat te learen, om dysels te ûntwikkeljen.
No, ik bin op sich wol leergierig, ik stean wol iepen foar in nij, foar in nij yts. It is allinnich uh, it is natuerlik wol in puzel, wêr't we it allegear oer hân ha, en bern en ynkommen en foar iderien soargje en dan ek noch in oplieding, dus ja, ik fyn learen seker belangryk, mar it is even, ja, gean we it, gean ik foar elkoar krijen sis mar.
Ja, dat fynst spannend. As it yn dizze kombinaasje allegear slagget.

Want it is belangryk om ergens te kommen, om wat te learen en om, hè, om je dêrfoar yn te setten en om dan ek wat fierder te kommen yn de maatskippij.

En uh, ja, ast sels neat leard hast, dan uh.
Ja, goed voorbeeld doet volgen, sizze se dan.
No, bijvoorbeeld.
Ja, nee, kloppet. Dus ja, ik fyn learen seker belangryk, ek as foarbyld foar de bern. Ik sit even te tinken oan myn mem, mar dy hat ek net echt uh, in oplieding, dy komt ek út de hoareka en dêrtroch, ja.
Wurket dat foarbyld foar dy ek wer.
Ja, ja. Dan net yn 'e kroegen, mar dy wurke yn in restaurant, mar ja, dêr wie ik as lyts famke ek altyd wol uh, beuzich, en no ja, sa der wat yn rôle sis mar.

Ja, ja, seker. Ja.
En uh, even sjen, hear. Do seist dat, dat ûnderwiis dy sa moai talike. Dêr woest, dêr woest wol wat fierder yn. En uh, no, in oare fraach fan my is fan uh, wat fynsto belangryk om dyn eigen bern mei te jaan?
Uh, bliuwe praten oer dyn gefoelens, gean it net ûnderdrukke of ynfolje mei wat oars, dus ik tink dat dat wol in hiele belangrike les is wat ik se meijaan wol. Ja, en toch ek, ja, bliuwe learen, sa lang't it kin. En uh, gean echt earst oriïntearjen watst wolst en net mar freondintsjes achternei rinne omdat dy tafallich ek dat dogge. Ja.
Dus eigentlik wolst se in bytsje behoedzje foar de fouten dy'tst sels makke hast.

Ik tink dat in hoop memmen, of âlders yn ieder gefal, dat hawwe. Mar ja, seker, dêr soe ik se graach foar behoedzje wolle, ja. Ja.
Hast in rydbewiis?
Uh, ja, mar dy is uh, ja, nee. Nee.
Nee. Mar do hast in wol in rydbewiis, mar do hast it net?

Mar dat, uh, dy perioade giet toch ek wer in kear foarby? Datst hast?

Ja, ja. Dus ja.
Kenst dus al ride, mar ja, dan moatst wer opnij rydles hawwe, dat kostet natuerlik in protte jild.
Seker, ja. Ja, ik ha gewoan in rijontzegging krigen toen. Dan moatst gewoan dyn hiele teory en de lessen en it eksamen, it giet natuerlik wol yts sneller omdat ik it natuerlik oait al helle ha, mar ja, dat is ek in flinke kostepost. En no skeelt it dat we alles yn it doarp tichtby ha, dus ik kin alles op de fyts dwaan. Mar in autorydbewiis is natuerlik wol maklik.
Ja. Mar dat sit der even op dit momint net yn, begryp ik wol.

Dêr sit noch wer in útdaging om dat wer op 'e rit te krijen.
Ja, ek noch, ja. Seker.

Ja, no ja, in útkearing eigentlik foarnaamlijk, en ik krij wat hiertaslach en ja, it is gjin fetpot, mar uh, ja.
Do kinst it der krekt fan dwaan?
Ik kin it derfan dwaan en uh, ik kin mysels ûnderhâlde en no ja, ja, ik ha in ferslaving, dat kostet ek in hoop jild en dat kin ik ek finansiere op ien of oare manier.
Dat kin allegear fan in útkearing?
Uh, ja. Ja, ja. En myn mem dy helpt my wat mei it hûs, kwa fêste lêsten en ik bin mar allinnich, dus kwa boadskippen hoech ik ek net in gek soad. As je in hoop brûke, dan ite je ek net safolle, dus uh.

Mar uh, ik tink fan hè, do seist, ik ha in útkearing en ik kin my der krekt sa'n bytsje fan rêde, mei wat help fan ús mem mei de fêste lêsten, mar ast no beide bern wer yn 'e hûs hast, hoe sjochst dat dan foar dy?
No ja, mominteel net. Dus dat is ek echt wol in reden dat ik dus yts wer dwaan wol op it gebiet fan in oplieding of in wurk- en learyts, dat ik ek wer gewoan myn eigen sintsjes gean fertsjinjen, want ik kin mominteel net myn eigen bern en gesin ûnderhâlde.
Nee, dêr hast gewoan de finansjele middels net foar.
Nee, nee. Der moatte echt wol meardere stappen set wurde, wol ik de bern sis mar wer thús ha.

Uh, no, fan de earste, dêr ha ik in relaasje mei hân fan trije jier. Jier en dat wie in geplande zwangerschap. we woene. Mar ja, op it momint dat de âldste wie, in soad rúzje, en ja, hy wie gewoan eigentlik helemaal net klear om heit te wurden, dus dy hat, ja, fan de iene op de oare dei eigentlik syn spullen pakt en is fuortgien. En by de twadde, ja, eigentlik yn it hiele, want toen brûkte ik ek al, op in wylde jûn swanger rekke en besletten it te hâlden en. En ja, eigentlik heit helemaal net yn byld. Ik ha him wolris witte litten dat ik yn ferwachting wie, mar ja, hy hat wol hieltyd gelyk sein dat hy dêr niks mei te meitsjen woe hawwe.
En it binne beide Nederlânske jonges?
Ja. Ja. Mar net yn byld, dus. Nee, dy ha dêr bewust foar keazen ek.
Mar, en hoe wie dat foar dy?
Ja, dat is natuerlik wol pittich, ek omdat ik sels net op bin groeid mei in heit, dus dat wolle je bern eigentlik it leafst dan wol, mar ja, dat is my net slagge. En dy earste, fan myn âldste sis mar, dat is ek gewoan pynlik want it wie in relaasje en ja, yn myn beleving hiene we it hiel goed, dus dat is ja.
Ja, dat fielt dan ek wol as in ferlies.
Bijna in soart rouproses, ondanks dat de relaasje beëinige Ja. Ja, en ja, de twadde heit dat is natuerlik ek in schrijnend ferhaal, dat it dan ja, per ûngelok, is ek net per se in leafdefolle, stabile basis om natuerlik in bern op de wereld te setten.
Nee. En beide kearen hast de swangerskippen dan, no, nee, de earste kear wie dyn freon noch wol yn byld.

En wiest troud? Of net?
Nee, nee. Nee, nee.
En de twadde kear, toen wiest der gewoan helemaal mei. En do hiest ek al in berntsje.
Ja. Mar toen wie myn mem der gelokkich in hoop, mar ja, it is wol pittich, ja.
En toen dy twadde kear, toen seist, in wylde nacht, en middelengebrûk. Tidens dy swangerskip brûktest dus blykber ek it nedige?
Ja. Ja, en dat wie by de earste ek sa.
Toen ek al?

Wylst sa'n fijne relaasje hiest.
Ja, no ja, hy wie krekt sa fout as ik sis mar, dus wy lutsen elkoar dêryn mei en dan giest it op in gegeven momint ek normalisearjen en bagatellisearjen. Dus ja, wy brûkten beide, ja.
Jim hienen it moai, mar jim brûkten allebeide.

En uh, hoe wie dat toen by de befalling? En mei dat berntsje? Want ja, dêr wurde je altyd hiel bot foar warskôge, om fan alles en noch wat te brûken wat net sûn is en mei ferslavingen dan ek sa is.
Ja, kloppet. Ja, de âldste dy hat der ek echt wol, ik moat even neitinke hoe't dat ek alwer hjit, as je alkohol en drugs brûke yn 'e swangerskip, momint. Ik sjoch dij ek skriuwen, blurren.
Uh, ja, kin aansten.

Ja. Ik sit even te sjen wat dat allegear, uh, ja, no ja, by beide, se wiene beide hiel lyts, dus uh.
Te leech geboartegewicht.

En roken hat der ek noch ynfloed op natuerlik.
Ja, ja, en roke ha ik echt wol, ja, it gebrûk, ja, wol minder dan dat ik normaal die sis mar, mar echt wol noch wol maandelijks, mar roke dat ha ik gewoan altyd daagliks dien.

Even it alkoholsyndroom opsykje. Hjit it alkoholsyndroom?
Ja, hoe hjit dat ek alwer?
Ja, it hat echt in uh, ja.

Ja, FAS hjit it.
Ja, dat is ek sa. Ja, mei in f.
Ja. Even sjen. Oh ja, de bern hawwe ek bepaalde kenmerken yn it gesicht, dus uh, de âldste hat hiele smelle eagen en hiele dunne bovenlip en in platte noas. En neurologysk, ja, de jongste hat gewoan in hoop gedrachsproblemen ek, ja. En dy is noch mar trije, mar dy komt gewoan net tot spraak en uh, is in soad boas en verdrietig en, ja.
En, no ja, do seist, ik hâld in protte fan myn bern en ik soe hiel graach wolle dat ik se sels wer by my hie, mar watst no omskriuwst, dat is eigentlik wol hiel slim en dat is ek yts dat gewoan net tydlik is, mar dat gewoan levenslang is, hè.
Ja, kloppet, ja.
En uh, wat dêr faak ek begelieding by nedich is, om dat yn goede banen te lieden, om sokke bern uh, ja, dy kinne soms ek helemaal net selsstannich leve, dy ha sels ek altyd begelieding nedich.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

Ja, seker. Ja, dan sil ik ek yn gesprek moatte mei in pedagooch dy't mei my meisjocht yn 'e opfieding.
Ja, dat tink ik wol, ja. En it soe, se binne no by in pleechgesin, en dat pleechgesin, dat kriget wierskynlik ek begelieding om mei dyn bern om te gean. En uh, ja, miskien soest, as de bern, asto safier bist dat de bern wol by dy wêze kinne, dan soest miskien ek noch in pleechgesin ha kinne dêr't se yn it wykein binne, om dysels in bytsje lucht te jaan om dit fol te hâlden, want dit is in enoarme opgave.

Ja, der binne ek sokke mooglikheden foar wykeinpleechsoarch.

En uh, dat is ek om de âlders wat lucht te jaan, sadat se, no ja, de bern langer sels opgroeie litte kinne by hun thús, hè, want oars moatte sokke bern ek wol nei in ynrjochting. No ja, om dêr no je bern levenslang te hawwen, dat is ek net fijn. Dus uh, dêr soe ek noch oan tocht wurde kinne. Hè, mar it is dan wol in ferhaal fan dyn eigen leven op 'e rit krije. Op ferskillende spoaren, hè, mei earst it oanpakken fan de ferslaving en it krijen fan begelieding foar dysels, want do seist, no ja, dêr ha we it eins noch net sa bot oer hân, do seist, je brûke dit natuerlik ek net foar niks. Hè, dat hie ek in achtergrûn, datst dat diest.
Ja, seker.
Wolst dêr noch wat oer fertelle?
No ja, ik tink dat der in hoop sit yn myn, ja, it net opgroeien mei in heit wellicht. Bepaalde dingen dy't ik mist ha, uh.
Wat mistest dan?
Ja, witst, myn mem wie echt fantastysk, mar sa'n vaderfiguur, en ja ik fyn it ek muoilik om dat ûnder wurden te bringen omdat ik natuerlik noait in heit hân ha, mar uh, ja, gewoan in stabile, rêstige faktor en uh, ja, dat. En de oaren hienen dat wol en ik hie dat net. Dus uh, ja, en dan op 'e middelbere skoalle natuerlik gau stopt mei skoalle en dan komme je eigentlik in bytsje mei de ferkearde minsken en je probearje it in kear en dan, ja, is it ferdôvjen toch ek wol lekker en maklik en no ja, foardat je it witte binne je ferslave.
Ja, ja. Ik moat even werom, even wat frege ik dy. Oh ja, oer de achtergrûn, hoe't it kaam wie datst, dat it middelengebrûk by dy taslein hie sis mar. Ja, dus eigentlik it fertriet omdatst sûnder heit opgroeid bist en datst dêr gjin kontakt mei hiest. En uh, no ja, as je op in gegeven momint nei skoalle, as je dêrmei ophâlde en je ha net safolle om hannen en je sitte net echt tusken de goede minsken.
Nee, en de hoareka en in bytsje yn de drugsscene eigentlik.
Ja, dan komt fan it ien it oare.

En foar't je it witte, dan kinne je der eigentlik net mear sûnder.
Nee.
No ja, goed, dat soe dan eigentlik op 'e rit moatte. Do bist dêr no hiel gemotiveerd foar, hear ik wol. It is in, hè, net maklik trajekt.

No, en do bist ek motivearre foar in nije oplieding, dêr hast echt wol sin oan ek. En hast ek motivaasje fan binnen út, hè, do wolst ek wat foar dyn bern betsjutte en in foarbyld foar harren wêze, fan dat is belangryk. En uh, no ja, stel je voor datst, datst wer wat wurk krije kinst op dyn eigen nivo, dan komme der ek wat mear sinten binnen as allinnich fan in útkearing.

Dat soe miskien kinne, bijvoorbeeld, ast inderdaad ek al tidens dyn stúdzje ek alwer wat mear fertsjinje kinst, dat soe wol hiel moai wêze. En ik tink dat it allegear wol, no ja, net sa'n saak is fan de vlieg op de zolder, do moatst stapke foar stapke, hè, ek mei de bern, it binne bern mei in rêchsek, dy ha no fan alles mei makke yn hun jonge leven en se ha net in goede start hân, troch dyn middelengebrûk. Dus dat liket my ek wol hiel, ja, fielst dy miskien ek wol, hè, ferfelend oer.
Ja, dat is ek in bepaald skuldgefoel dêr'tst mei kampst natuerlik, ja. Dat, ja, der binne bepaalde dingen, dêr komme hun noait wer fanôf. En ja, dêr koenen hun net safolle oan dwaan.
Sy kinne der niks oan dwaan, hè. En, ja, sy moatte hun leven liede mei de gebrekken dy't se dêrtroch, troch dat feutaal alkoholsyndroom ha, en dat is net maklik.

En do moatst dermei omgean. En uh, no ja, se sitte no yn in pleechgesin dat dat hantearje kin, en uh, as der, stel je voor, it soe moai wêze as der kontakt komme koe, dat se sjogge datsto helemaal fan plan bist om dyn leven op 'e rit te krijen, en datst it fertrouwen krijst om ek wer ris mei dyn bern yn kontakt te kommen, dat dy relaasje tusken jim wer ta stân komt.
Ja, dat soe hiel fijn wêze.
It is in meerjarenplan, tink ik.
Ja, en dat op myn fiventweintichste.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

Dêr bin ik bliid foar.
Hast dan ek noch fragen, oare fragen oan my?
No, ik tink dat wy aardich alles hân ha. Wêr't ik no hinne moat, myn ferfolchstappen kwa oplieding of wurk, uh, ja.
No, ik moat ynienen tinke oan ek, no, dit binne allegear wol hiele serieuze, drege dingen, hè, minsken wolle ek wolris even wat oars, en hast ek noch freonen, dêr'tst wat oan hast? Of dy't wat foar dy bestjutte kinne? Dy't dy steune kinne?
No ja, myn freonen dy sitte eigentlik yn deselde ellinde as ik, as it giet om drugsgebrûk.
Oh. Dat is net echt in opsje, om yn dat netwurk troch te gean.
Nee, nee. Dan moat ik echt by myn mem en by myn broer wêze.
Ja. Mar is der ek in mooglikheid datst wat oarssoartige freonen fynst?
Ja, miskien moat ik wat gean sporten ofsa. By in tennisvereniging ofsa.

Ja, dêr wat minsken.
In leuke tennislearaar oan 'e haak slaan.

Ja, bist meager genôch. Hoechst it foar de lijn net te dwaan.

Ja. Ja, in bytsje, inderdaad, de sosjale kontakten, lekker ek even it hûs út.

Ja. Ja, no, dat is wol sa.
Earst mar nei de hûsarts.
Earst nei de hûsarts, dat is it earste dat dy te dwaan stiet.

En it is wol, wol belangryk datst sels ek in soart stip op 'e hoarizon hast, want soest it sels ûnder wurden bringe kinne? Watst, wêr'tst no úteinlik graach útkomme wolst?
No ja, ik wol graach fan de ferslaving ôf en myn bern wer thús. Dat is eigentlik prioriteit nûmer één. Mar goed, dêrby komt sjen dat ik dus ek graach wer yts wol dwaan wêr't ik echt blij fan wurd op it gebiet fan wurk. Uh, no ja, en ik fyn toch eigentlik dy tennisklup ek wol in hiele leuke.
Datst dêr, ja, om wer wat leuke kontakten op te dwaan.

En miskien ek wer in relaasje, wit ik net?
No, lit dy mannen mar even sitte.
Earst mar even net.
Earst mar even de bern en dan komt dat wellicht oait wol wer op myn paad, mar dêr moat ik no net oan tinke, nee. Earst mysels mar even.
Measte wol hân, hè?